Goeiemiddei.
Goeiemiddei.
Jo hiene even skille, hè, want jo woene even wat sjen litte, hè?
Ja, ja. Ik ha hiel erch lêst fan de rjochterfoet, uh, sinds justermiddei. En ja, it is in bytsje swollen. Ik ha wol lêst fan

Ja, it jout in bêst wol swier gefoel eins en it ferkleuret ek, it is in bytsje read, dus ik tocht, ik belje mar efkes.
Ja. No, goed dat jo even skille ha. Want jo sizze fan no, ik ha lêst fan 'e foet. Uh, en bedoele jo dan de hiele skonk of bedoele jo allinnich it kút of de foet yn ingere sin?
Foaral de foet, ja. Eins allinnich de foet, ja. Ja, en ja, ik ha dêrneist wol in bytsje in ferhege temperatuer. Uh, ik ha him metten mei de termometer en doe kaam ik op achtentritich en in ien. Achtentritich punt ien. Uh, dus dat derneist. Mar ja, it is wol foaral de foet.

Ja, ik ha twa jier lyn, ha ik tromboaze earder hân.

No, ja, eins wol, ja. Ja, ik ha wer it sear by it opstean, ha ik wer lêst fan. En it rinnen natuerlik, ha ik ek, dat docht ek wat sear. As ik stilstean, dan is de pine wat minder. Uh, mar ja, ek dat it sa swollen is en dat it wat read is, dêrtroch tocht ik fan it soe bêst wol wer tromboaze wêze kinne.
Ja, ja. Dat soe hiel goed kinne, hè. Mar wol hiel ferfelend.

Want wie der doedestiids ek in oanlieding, dat jo dy tromboaze krigen?
No, ja, ik ha wol in tiidsje rookt. Ik ha in tiidsje rookt, mar ik bin wol stoppe no. Uh.
Hiel goed, dat is in goed ding.
Ja, absolút. Mar ja, dat dus foaral.
Oké. Want ik sjoch hjir ek yn jo dossier dat jo, hè, dat twa jier lyn, toen wiene jo ek operearre.

Uh, ja. Eins wol. Ik ha wol famyljeleden dy't der ek lêst fan hân ha.
Oh ja.

Allinnich tromboaze of ek wol longembolyen?
Uh, ja, beide eins wol.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

No, ja, ôfrûne wike dus.
Oh, ôfrûne wike.

Oh, oké. Oh ja, dêr hie ik noch gjin brief fan krigen. Oh, wat ferfelend.

Ja, inderdaad, ja.

Ik koe dus in tiidsje efkes net rinne.

Inderdaad, ja.
Ja. Oké. En uh, hiene jo koartlyn ek noch reizen makke yn it vliegtuig of lange busreizen foar safier?
Uh, nee, dat eins net, nee.
Dat net, oké. En dus mear de operaasje, hè?
Ja, ja. Ik ha ek in kantoarbaan, dus ik sit bêst wol in soad ek stil en achter myn, achter myn buro. Allinnich ja, miskien wat te stil. Want no ha ik wol hiel erch lêst fan myn foet.
Ja. No ja, jo koenen natuerlik net sa goed rinne, hè, troch dy, troch dy operaasje. En no, ik tink, hè, want uh, hienen jo tidens de operaasje ek noch medisinen brûkt, bloedfertinners bygelyks?
Uh, ja, dy ha ik wol, dy ha ik wol hân, ja.
Oh, ja. Oké. No, dan is it ekstra ferfelend dat der dan toch wer ferskynsels binne fan eventueel, hè, in tromboaze. Mar ik tink dat we, hè, noch mar even sjen moatte, hè, hoe't de foet, hoe't de skonk derút sjocht.

Hè, en ik wit net, woene jo der noch wat oan tafoege?
No, ik wol eins in ûndersyk dwaan eins.

Ja, seker. Hè, want dat wolst earst, no ja, dan moatte je eigentlik ek wer noch oare medisinen ha.

Hè, om te foarkommen dat jo in komplikaasje krije. Hè, fan de tromboaze. Hè, want ien fan de komplikaasjes kin wêze, hè, dat jo uh, ek in longemboly krije, hè, dat der sa'n stolseltsje, hè, fanút de foet yn 'e bloedbaan, hè, nei de longen giet. En dat is natuerlik wol in wichtich, hè, en earnstige komplikaasje. Dus we moatte der alles oan dwaan om dat ek te foarkommen fansels, hè.
Fansels, ja. Ja, ik wol ek net dat it noch in kear yn 'e takomst, dat ik it noch in kear yn 'e takomst krij.

Nee. No, ik tink dat we earst mar even sjen moatte, hè, oft der yndied dêrfan sprake is. Hè, dus dat behelst eins twa dingen. Earst in lichaamlik ûndersyk en dêrnei kinne we ek noch even bloedprikke, hè, mei in fingerprikje. Uh, en dan wurdt in bloedwearde bepaald en dan kinne we sjen wat de, hè, kâns is op in tromboazebeen. En mocht dêr wol in fertinking op wêze, hè, dan gean jo even nei it sikehûs, nei de röntgenôfdieling en dan sille se dêr mei in echo sjen, hè, oft dat inderdaad ek it gefal is.

Dat soe hiel bêst kinne.

Hè, dan meie jo de lange broek wol even útdwaan en op de ûndersyksbank plaknimme en dan, dan sil ik it even, it ûndersyk dwaan.
Hielendal goed, dankewol.
Graach dien. Kom mar mei. Zo, oké. No, ik sjoch inderdaad, hè, dat jo ien skonk, hè, dat benammen it kût, dat dat wol wat tsjokker is. Hè, as it oare. Ik mjit it ek even op. En dan mei in mjitlint. No, dan sjoch ik dat de iene kant is ienentritich sintimeter en de oare kant is fjouwerentritich sintimeter. Dat is dochs wol in goed, in grut ferskil. Hè, en it is ek bêst, bêst wat read en in bytsje glei. Hè, it glânzet in bytsje, de foet. En as ik myn hân derop lis, hè, dan is it ek wol wat waarmer. Hè, as ik de iene kant fiel, is it waarmer as de oare kant.

En ik druk ek noch even myn tomme deryn, om te sjen oft der noch wat focht yn 'e skonk sit. No, dat is net it gefal. Hè, dus ik tink toch wol, hè, dat de kâns dat it in tromboaze is, hè, dat dy toch wol, uh, toch wol grut is. Hè, ek omdat der gjin oare dingen oan 'e hân binne. Hè, ik sjoch noch wol even it lidteken, fan wêr't jo operearre binne. Mar dat, hè, dat is net de oarsaak fan de klachten dy't jo no ha.
Nee. Oké, hartstikke moai. Moat ik dan ek wer in steunhoas drage? Want ik draach no al ien, mar ik wit net oft dat wol helpt.
Nee, no yn earste ynstânsje, hè, we moatte natuerlik earst even in diagnoaze befêstigje. En uh, hoazzen, hè, dat is goed om de earste tiid te dragen. Hè, as de diagnoaze der is, hè, dan gean jo wol eventsjes nei in uh, ien dy't foar jo de hoazzen even op maat oanmjit. En dan is it goed om de earstkommende tiid, hè, dy hoazzen even oan te hawwen. Dy hoege jo allinnich oerdeis oan te hawwen. Nachts kinne se út. Hè, en dan nei in pear moanne, sjogge we eventsjes, hè, uh, oft jo se noch nedich ha. Hè, want se binne eigentlik foaral bedoeld foar de, foar it swollen fan 'e skonk. En net sa sear ek om it te foarkommen. Hè, en omdat jo it no twa kear hân ha, moatte we ek wol even sjen, is it miskien net in idee, hè, dat jo wat langer noch dy bloedfertinners brûke, of dat jo dêr oer in pear wike dochs wer mei stopje kinne.

No, dy soargje derfoar dat it bloed wat minder snel stolt. Hè, sadat der net fan dy stolseltsjes yn de bloedfaten komme. Hè, dy't it bloedfet ôfslute of dy't in reis meitsje kinne troch de bloedbaan nei de longen bygelyks.

Ja. Ja. En ja, wat binne de risiko's eins? Dêr sit ik wol oer yn, de risiko's fan tromboaze.
No ja, it wichtichste risiko, hè, dat ha ik al even neamd. Hè, dat is dat jo, hè, in longemboly ûntstiet. Dat is natuerlik in libbensbedriigjende situaasje. En fierders, ja, jo kinne der ek wol wat lêst fan hâlde, hè, dat jo wat faker in swier gefoel yn 'e skonken ha. Hè, of uh, dat it wat, ja, wat minder prettig oanfielt. Hè, mar it wichtichste risiko is eigentlik dy longemboly. Dêr binne we wol benaud foar, hear.

Oké. No, tankewol, dan.

Graach dien. Ik hoopje dat it wat antwurd jûn hat op jo fragen, hè, en uh, op de ûngerêstheid.

We sille sjen wat we deroan dwaan kinne, hè.
Ja, no, dat helpt my hiel erch, tankewol.
No, graach dien.